Ja.
Uh, goeiemoarn. Sis it ris.
Goeiemoarn. Ja, ik ha dus, ik ha sûnt in wike, ha ik lêst mei pisjen en ja, dat is wol ferfelend want it, ja, docht hieltyd ek mear sear, en ik moat ek faker nei it húske. En dan komt der ek hieltyd minder út.
Ut. Oh, wat ferfelend jong. En uh, dat spilet al in wike?
Ja. Ja, en ik tocht fan no, it falt noch ta en dat, ja, ik wit it net, miskien ha ik wat ferkeards iten ofsa of wat te folle dronken, mar ik ha dus echt no, ja, der siet sûnt twa dagen ek noch wat bloed yn, dus ja, no meitsje ik my echt wol soargen.
En uh, wêr bist bang foar as ik freegje mei?
No ja, want ik ha dus myn, myn heit, dy is dus hiel jong ferstoarn oan de prostaatkanker, dus ja, dêr bin ik wol wat bang foar, dat ik dat miskien ek ha, want ik ha ek wolris heard dat dat erflik is, of dat dat miskien yn 'e famylje sitte kin, dus ja. Ja.

Ja, hy wie dus noch krekt fyftich, dus dat is echt wol.
Oh, dat is wol hiel jong inderdaad.
Ja, dat is fierstente jong, ja.
Ja. En no bisto noch mar achttjin, uh, ik ha noch noait meimakke dat ien fan achttjin prostaatkanker hie. Uh, en út ûndersyk blykt ek net dat dat in erflike aandoening is gelokkich.
Oh, oké.

Mar goed, witst, as it dy gerêststelt, dan kinne we prima in kear in PSA prikke. Net op dit momint, uh, want de PSA, dy giet omheech by prostaatkanker, mar ek by in ontsteking fan de prostaat.

Uh, mar faak sjogge we by mannen, as dy in blaasontsteking ha, dat dy prostaat ek in bytsje meidocht en uh, dus dan moatte we eigentlik earst dy ontsteking opromje. En dan kinne we in PSA prikke om te sjen fan hé, wat is der oan 'e hân? Want as we dat no dogge, dan ha we in kâns dat we in ferhege PSA ha.

Wylst der neat oan 'e hân is.
Nee, oké. Mar is sa'n ontsteking dan ek net slim?
No, dêr moatte we wol wat oan dwaan. Mar we moatte earst witte wat de oarsaak is fan dy ontsteking. Dus uh, as it goed is, hiest wat urine meinommen. Hiest dat al by de assistinte ynlevere?
Ja. Ja, dat ha ik al dien, ja.
Dat hast al dien. No, dan sil ik ris even by de assistinte hearre oft dêr al in útslach fan is. Dus, ja. No, de assistinte seit dat de útslach der is en dit is dúdlik in blaasontsteking.
Ja, en wêr kinne, ja, wêr kinst dat oan sjen dan? Want ik uh.
Uh, no, as wy sis mar, wy ha in testje, dy dogge in stickje yn 'e urine en dan sjogge we nei, sitte der wite bloedlichaampjes yn, sit der bloed yn? Uh, no, we sjogge ek nei nitryt en nitryt is in stofke dat troch bepaalde baktearjen makke wurdt dy't faak in blaasontsteking feroarsaakje. En uh, no wie dyn nitryt uh, dy wie net posityf mar oan 'e wite bloedlichaampjes en it bloed koene we dúdlik sjen dat dit wol in blaasontsteking is.

No, sa't ik krekt sei, sjogge we faak by mannen en jongemannen sa as dysels, dat as der in blaasontsteking is, dat dy prostaat meidocht. Sjoch, ik ha hjir in plaatsje, as we dy yn twaën hakke, dogge we net, mar dan sjocht it der sa út. Dan ha we hjir de blaas. Dan ha we de urinelieder en dy giet troch dy prostaat hinne.

En dan giet er sa nei bûten ta.

Ik soe graach ûndersykje wolle oft dy prostaat meidocht, dat is in wat ferfelend ûndersyk, uh, want dan wol ik oan 'e prostaat fiele. No, en sa'tst hjir op it plaatsje sjen kinst, uh, fia de anus kin ik goed by dy prostaat komme. Uh, no giet dat ûndersyk it alderbêst asto op dyn hannen en dyn knibbels sitten komst en dan gean ik mei ien finger even fielen. It goede nijs, ik ha hiel lytse hantsjes, dus uh, ik ha ek mar lytse fingerkes, dus it, it fielt faak net noflik, mar we sille sjen.

Uh. As ik sa fiel, docht dit ek sear?
Ja, dit docht wol sear, ja.

Ja, ik ha dus thús ek myn temperatuer al metten en doe kaam ik út op sânentritich komma acht graden, dat is wol wat in ferheging.
Ik soe krekt sizze, hy is hjir sânentritich njoggen, dus dat is inderdaad ek wat ferheging.

Uh, en dan wol ik noch even op 'e rêch slaan.

Docht dit ek sear?

Yn 'e rêch, ja. En makket dat noch ferskil, links of rjochts?
Uh, nee. Nee, net echt.
Net echt. Goed. Uh, no, as ik uh, dit sa sjoch sis mar, dan hast in blaasontsteking mei in prostaatontsteking, wy neame dat in prostatitis. Dat is ontsteking fan de prostaat. Uh, en dêr hast wat ferheging by. Ik tink, want we binne no noch yn 'e moarn, dat dat jûn wol echt koarts wêze sil, want ik gean derfan út dat it boven de achtentritich komt dan. Uh, do bist achttjin jier. Bist ek seksueel aktyf?
Uh, nee, noch net echt.

Nee, goed. No, dan hoege we net oan in soa te tinken.

Want dat is wol faak in oarsaak, kin in oarsaak wêze fan dizze klachten.
Oké. Ja, want ik, ja, ik begryp ek dat dit by froulju ek folle faker foarkomt en ik bin fansels in man, dus ik, ja, ik freegje my wol ôf fan wêrom ha ik dit dan no ynienen.
Ja, pech. By froulju is it inderdaad, dy krije folle makliker in blaasontsteking want sa´t ik dy op ´e plaat sjen lit, dyn urinelieder is frij lang. By frouwen is er folle koarter.

Uh, mar by mannen kin dat dus ek gebeure. Uh, omdat dyn prostaat meidocht en omdatst wat ferheging hast, betekent dat wol dat we wat langer behannelje moatte.

Dat betsjut datst, do krijst fan my in kuer fan twa wiken. Twa kear deis in pil. Uh, en uh, dat, dy ha wol wat bywurkingen. Kinst der wat diarree fan krije.

Faak falt it wol in slach ta mei de diarree, wurdt it foaral wat tinner. Uh, as it dy echt de hiele dei by de hakken del rint, dan meist in diarreeremmer nimme, mar leaver net.

Dy wurket net minder goed. Uh, mar uh, it is sis mar alles wat der gebeurt, dat, it is net foar niks dat it derút komt. Dus we wolle dat leaver ek net te bot opstopje.

Uh, dus leaver gjin diarreeremmers, mar as it te bot giet.

Dan mei it wol, de kuer hat dêr gjin ynfloed op.
Nee, oké. Nee, dat woe ik witte, ja.
It is wol belangryk, dizze kuer mei net mei molkeprodukten ynnommen wurde.

No, by it nimmen fan de pil sawiesa net, mar freegje it even by de apoteek. Ik miende dat der twa oeren om de pil hinne, datst gjin molkeprodukten ha meist. Mar dat wit ik net seker, mar dat binne dingen dy't se by de apoteek goed witte.
Ja, dat is wol moai.
Dus freegje by de apoteek even fan mei ik tuskentroch wol molke ha? Want ja, ik, twa wiken gjin molke, dêr moat ik trouwens ek net oan tinke.

Dat is wol hiel lang.

Dêrom tocht ik ek fan ja, dat.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
En wêrom is dat?
Uh, omdat sa'tst seist, by frouwen is it hiel gewoan dat se in blaasontsteking krije, by mannen wat minder gewoan. Dus dan wolle we wol graach witte, ek omdatst twa wiken behannele wurde moatst, wol ik wol graach witte, hast de goede kuer?
Ja, oké, en.
Want it is in bytsje sonde datsto twa wiken pillen slikke moatst en as dy neat dogge en uh, mei sa'n kweekútslach ha ik binnen fiif dagen de útslach.
Ja, dêrom. Mar kin ik dan no al wol begjinne mei dy kuer, of?
Ja, want sis mar, ik sykje in kuer op, dy uh, wy ha safolle baktearjen en sis mar dizze kuer dy pakt sa'n stik, dus dy pakt njoggentich prosint, dus we ha tsien prosint kâns dat we mis sitte. Uh, dus dêrom dogge we dy kweek, dan witte we it seker.
Ja, ik begryp it.
Mar uh, dan, ik gean der eigentlik fanút, no, dat we mei dizze kuer de goede te pakken ha.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
En dan meitsje ik in formulier foar dy, foar it bloedprikken. Uh, en dan nei dy kuer sis mar, uh, ûngefear twa dagen nei dy kuer, dan meist even bloedprikke, want dan gean we derfan út dat dit probleem oplost is. En dan sille we sjen nei dyn prostaat, mar dêr ferwachtsje ik dus gjin gekke dingen fan.

Ja, en ik hie noch wol in oare fraach, want ik ha dus in allergy foar nuten, ja, it is fierder net deadlik ofsa, mar wol, ja, ik ha dat wol in bytsje, en ik ha dus uh, ja, ik tink njoggen dagen lyn ofsa, ha ik by fersin wol nuten binnenkrigen. En ja, ik tink wol fan ja, twa dagen letter begûnen dy, dy klachten, dus hat it dêr ek wat mei te meitsjen, of soe dat kinne? Of is dit gewoan echt tafallich?
Dat is echt tafal. Sis mar, ik kin dêr absolút gjin ferbân tusken fine.

Oké, dat is ek moai.
Dus dat, dizze kuer kin feilich by in notenallergie.
Ja. Ja, en dat apoteker wit it ek, dus dat is.
Dy, ja hear, dus dy hâldt it ek allegear yn 'e gaten.
Ja, oké. Nee, dat is moai. Want nee, ik ha dat soms wol, dat ja, ik besykje it fansels wol te foarkommen, dat dat bart, want it is net, net goed om te folle nuten te iten dan, mar ja, soms dan bart it dochs by fersin en ja, it is wol goed om te witten dat dat, ja, de klachten dêr dan yn alle gefallen net mei te krijen hawwe.
Nee, seker net.

Ja, dat is it wol. Ja. Ja, tankewol.